en dan kinne we wol begjinne. No, goeiemiddei. Wat noflik dat jo my even te wurd stean wolle. Uh, ik, ja, ik moat sizze, ik ha in soad lêst fan pûsten de lêste tiid. Uh, ik ha lêst fan reade en jokjende eagen en uh, ek wolris wat jokte op 'e hûd. It sykheljen giet somtiden wat dreger, dan krij ik it ek wat benaud en no ja, ik, ik hie it ferline jier al en dit jier is it wer weromkaam. Uh, fanôf de maitiid eigentlik.
Fanôf de maitiid.

Ja, nee, wat ferfelend dat jo dêr lêst fan hawwe. En foarrich jier is it ek rûn de maitiid begûn?
Ja, ferline jier ek yn 'e maitiid, dus it, ja, it wie dit jier wat earder as ferline jier. Uh, ferline jier wie it tink ik maart ofsa, en dit jier begûn it yn febrewaris al. It wie ek wat earder moai waar as ferline jier, dus no ja, dêr, ik wit net oft it dêrmei te meitsjen hat, mar dêr skow ik it dan mar wat op ôf. Mar beide kearen, ja, yn 'e iere maitiid.

Ja, yn 'e rin fan 'e simmer waard it wat minder, yn 'e maitiid wie it wol it slimst, mar yn 'e simmer hie ik it ek wol wat. Doe't, doe't it hjerstich waar, ja, doe wie it eigentlik fuort en yn 'e winter ha ik der hielendal gjin lêst fan hân.
Winter hielendal gjin lêst fan hân.
Nee.
Ja, dit, dit sjogge we wol faker. Dit, dit klinkt wol echt as in pollenallergy. Sjochst echt wol tusken febrewaris en, no ja, maaie ûngefear, dan komt it. En wat jo ek al sizze, it wie dit jier, yn it begjin wat moaier, moaier waar dan it jier hjirfoar. Dus dat hat der wol mei te krijen, dat de beammen de pollen loslitte en no ja, jo fange dy op en dat, jo lichem jout der in reaksje op. Uh, wy ha dêr wol wat foar, foar de, foar de, no ja, foar it soad prûsten ensa, dêr ha we wol medikaasje foar. Kin ik jo wol, wol foarskriuwe. Der binne ek wol dingen dy't je gewoan by de drogist krije kinne.
Watfoar medisinen binne dat dan? Moat ik dan, moat ik dan salve smarre of moat ik dan noasspray nimme of fan dy piltsjes?
Uh, je ha se yn piltsjefoarm en yn in noasspray. Uh, dy ha se beide. Der binne in hiel soad ferskillenden fan, uh, ik sil noch even sjen wat ik jo presys foarskriuwen gean. Uh, mar it measte kinne jo ek wol gewoan by de pleatslike drogist helje, dus dan hoech ik je sels net iens in uh.
Dat hoege jo dan net foar te skriuwen.

En dan skriuw ik wol even wat foar, dan krije jo, sa't dat hjit, corticosteroïden.
Want wat helje dy, wat helje dy medisinen út?

Oké, en histamine is dat stofke dat ik oanmeitsje yn myn lichem, of is dat?
Ja, dat is in stofke dat jo oanmeitsje yn jo lichem. Uh, en dat is in, it ymmúnsysteem makket it oan, dy sjocht de pollen as in yndringer, as in soart baktearje of in oar yts en dat begjint it oan te fallen. Uh, wylst dat hielendal net nedich is. Uh, ja, dêr kinne je net safolle tsjin dwaan, allinnich dat we de klachten wolle ferminderje. Uh, dus ja, earst probearje by de pleatslike drogist uh, dy piltsjes, ik skriuw it sa even op in papierke wat jo helje kinne. En uh, mocht it no sa wêze dat it mei uh, mei in wike as fjouwer, fiif, dat it noch net minder wurden is, dan moatte jo even wer weromkomme, dan skriuw ik even uh, wat oars foar, in oar salfke.

Uh, jo binne allergysk foar de pollen en dêrtroch krijt jo lichem in reaksje en dy reaksje, dat is dat histamine dat frijkomt, dus minsken dy't, no ja, jo ha dan lêst fan 'e pollen, mar der binne ek bijvoorbeeld minsken dy't lêst ha fan uh, fan huisstofmijt of fan uh, hûnen of katten, en dat komt, alle kearen komt histamine frij, mar it is in oar dinkje wêr't it troch frijkomt.
Ja, oké. Ja, want ik ha ek, ik ha ek wolris lêst as ik, no ja, pinda's of nútsjes ofsa yt, dan ha ik ek wolris wat lêst, dus ik tocht, ik bin hjir no, dus ik pak it fuort mar even mei. Mar ik tink wol dat ik dêr miskien ek wol in allergy foar ha.
Watfoar, watfoar klachten krije jo dan?
Ja, benammen it slokken giet dan wat dreech. Uh, ik krij der wolris wat útslach fan, mar benammen, ja, ek gewoan in lyts bytsje benaudens, dus. Dus ik mei bygelyks wol graach in sitkje bôle mei nútsjesmoar ite, mar uh, ik ha, no, ik ha altyd as ik dan oan it iten bin, dan sakket it hiel dreech nei ûnderen en dan, no ja, dan wurd ik der wat raar fan. Krij ik wat pinebealch, ik reitsje wolris wat oan 'e, oan 'e skiterij.
Begjint it ek wat te tinteljen yn 'e mûle?
Uh, jawol, ek wol.
Oké, ja, dat klinkt ek wol as in, as in lichte allergy foar, foar pinda's. Ik kin jo ek wol even trochferwize nei de ôfdieling immunology, en dan kinne se sjen wêr't jo, dan krije jo allegear plakkerkes op en oan 'e hân dêrfan, no ja, as jo dêr in reaksje op krije, dan witte se fan oh, diegene is dêr ek allergysk foar. Uh, dan kinne je ek sjen, dan dogge se foar allegear plakkerkes derop en dan moatte jo dat in pear dagen drage en dan sjogge se dêrnei ûnder dy plakkerkes wêr't jo allergysk foar binne.
Dan hoech ik dus gjin bloed te prikken?
Uh, se dogge soms ek noch wol bloedprikke. Uh, mar dit is wol de maklikste manier om te sjen fan no ja, wêr't jo presys allergysk foar binne.
Ja. Ja, dat soe wol noflik wêze, want ik fyn it strontferfelend.

En it binne fan sokke, binne der ek medisinen foar beskikber?
No, it belangrykste tsjin in allergy is it fermijen dêrfan, dat is eins stap ien. Pollen is frij lêstich te fermijen, je ha noch wol in, krekt as buienradar, ha je noch de hoaikoartsradar en dan, dy seit dan fan hoefolle pollen der ûngefear yn 'e loft binne en oft it dan bûten te wêzen is. Mar ja, pollen hielendal fermije, dat is wol hiel lêstich. Dus dêr jouwe we sneller medikaasje tsjin. Mar uh, tsjin no ja, de pinda's, dêr kinne jo, dat kinne jo wol fermije.
Ja, want ik lês ek wolris bygelyks, dat binne dan fan dy alternative genêswizen, uh, lês ik ek wol foar minsken mei heakoarts, dat it goed is om bygelyks huning te iten, uh, dêr't uh, in bepaald soart huning dêr't dan ek pollen yn ferwurke binne. Datst op dy wize eins in soart resistinsje opbouwe kinst.
Ja, datst it langsum opboust.
Dat, dat kin wol?
Ja, dat kin wol. Mar ik wit net per se oft dat ek mei dy huning ensa giet, sa fier sit ik net yn 'e matearje. Mar je ha dus wol, as ik jo ek trochferwiis nei de immunology, dan dogge se soms ek wolris, dan krije jo steeds fan dy prikjes mei dy allergyske stof deryn, wêr't je allergysk foar binne, en dan bouwe se dat hiel langsum op. En op in gegeven momint, dan hat je lichem der gjin reaksje mear tsjin. Dat kinne se dêr dan dwaan, dat dogge wy hjir by de húsartsepraktyk net. Mar dat kinne se dêr wol dwaan. Dus as ik jo dêrnei trochferwiis en sy dogge dy testen by jo en se sjogge dat it daadwerkelijk, no ja, wat it probleem is, dan kinne se dêr ek hiel gericht op uh, yts.
Mar sa wurket it mei, mei pinda's en nuten net? It is net sa dat as ik no stadichoan in lyts bytsje mear dêrfan iten gean, dat ik dan in resistinsje opbouwe kin.
Uh, it is ek wol gefaarlik as jo it sels dogge. Uh, want it kin wol wêze dat je, no ja, dat neame wy in anafylactische shock. Dat je wol, wat jo ek al sizze, fan ik krij it hiel benaud, dat jo luchtwegen helemaal slute en dat je helemaal gjin lucht mear krije. Uh, dêrom drage minsken dan ek wol in epipen, miskien wolris fan heard.

By hun. En dan kinne de luchtwegen, dy komme dan wer iepen te stean. Dan moatte je asnoch in ambulânse belje, dan moatte je noch nei it sikehûs ta, want je binne langer der allergysk foar dan dat dy epipen wurket, dus dat is echt in lêste rêdmiddel en ik soe it sonde fine as dat oait nedich is. Uh, dus ik soe it der net sels op weagje.
Nee, want je hearre wolris fan dy rare ferhalen, dat minsken mei in allergy, as se dat dan ite, dat se dan, no ja, út 'e tiid gean of noch slimmer. Tinke jo dat dat by my gau oan 'e hân wêze sil? Of, of falt it wol wat ta mei de allergy?
Uh, dat wit ik net. Dat doar ik no neat oer te sizzen. Uh, mar it kin wol wêze dat as jo der faker, it faker krije, dat it steeds erger wurdt. Uh, dus jo goaie eigentlik mei in, mei in dobbelstientsje yn 'e hoop dat it better wurdt, mar it kin ek slimmer wurde. En dat moatte we natuerlik net krije.
Nee, dat moatte we net ha.

Oké, dus jo sizze, ik moat nei in ymmunolooch.
Ja, dêr sil ik de trochferwizing foar stjoere. Ik skriuw sa even op in papierke welke medikaasje jo nimme kinne en wat jo dus by de drogist krije kinne. En mocht it no net better wurde yn 'e kommende fjouwer wiken, dan efkes wer weromkomme, even wer in nije ôfspraak meitsje, en dan sjogge we der wer even nei. En dan skriuw, kin ik jo wol wat foarskriuwe fia de apoteek.
En dat giet allegear automatysk? Of moat ik dêr sels ek noch dingen foar dwaan?
Uh, foar de, as jo oer fjouwer wiken noch wol lêst krije, dan moatte jo sels even foar in nije, nije ôfspraak.
En sa'n ymmunolooch, moat ik dêr sels noch achteroan?
Uh, ik stjoer de trochferwizing en dan krije jo kontakt fanút it sikehûs fan dy ôfdieling.
No, bêst genôch. Dan dogge we it earst sa.
Ha jo fierder noch fragen?
Nee, dit wie it wol.

Tankewol dokter.
Gjin probleem.